Goeiemiddei.
No, goeiemiddei. Ja, ik bin hjir, want ja, ik ha tink ik bêst lêst fan de gryp. En ja, dat is no al trije dagen sa, en yn it begjin wie it noch net sa slim, mar no sa as juster ek, toen wie it wol sa slim dat, toen tocht ik no, ik moat mar ris even temperatuerje want sa mâl ha ik it noch noait hân. En ik hie ek koarts, ik hie achtentritich punt seis graden koarts.

No, sa'n hege koarts ha ik noch noait earder hân.
Dit is de earste kear yn jo leven?
No, sa heech al, ja.
Oké, dat ha jo op sich wol netsjes dien op jo leeftiid.
Ja, ja. Mar ik ha ek net faak lêst hân fan gryp as ik hiel earlik bin, hear.
Nee. Mar wat ferfelend dat je je sa naar fiele.
Ja. It is slûch, wurch, mar foaral ek, no ja, in hiel soad pineholle. En ja, ek oer it hiele liif spierpine. Dus uh, en ik hoastje jonge. Ik hoastje my de longen út it liif. It is meast mâl.
Dit klinkt inderdaad hiel typearjend foar de gryp, ja, kloppet. Uh, en it is no trije dagen, sa sizze je.

Ja, ja, it is echt pynlik. It is tidens it hoastjen, nee, it is sa pynlik as wat. Neat oan. Ja.
En fanwegen it hoastjen, dan wurdt it ek natuerlik, dus dat helpt ek net mei. Uh, wat de hals oangiet, uh, mei it slikken docht it sear?
Uh, ja, net sa bot. Nee, nee, it sit foaral yn 'e luchtwegen. It is net sa sear yn 'e slokterm, nee, nee.
Nee, presys. En it hoastjen, sinds wannear is dat begûn?

Jo rochelje hiel wat ôf ha ik yn 'e gaten. Ja. Uh, en ha jo der sels ek al yts oan dien of dat noch net?
Uh, no ja, it is foaral foar dy pineholle, nim ik ris parasetamol en no ja, as de pine weromkomt, dan nim ik wer in piltsje. En sa ûnderdruk ik dat wat.
Dus dat nimme je allinnich as de pine dus opkomt.

Ja. Uh, de earste tip, dat jildt mei alles, mei de gryp, mar ek as je gewoan lêst fan 'e knibbel ha om myn part, nim dan fjouwer kear deis twa parasetamol. Dan bouwe je namelijk in pinegrins op, want oars dan geane je elke kear der krekt derûnder en dan moat je hielendal wer opnij begjinne om boppe de spegel te kommen.

Dat is no mei, ja, juster wie ik al aardich oan de parasetamol. Dus dat is mei gebrûk fan parasetamol.
Ja. Want sjoch, parasetamol werkt natuerlik ek temperatuerferleegjend.

Ja, soe kinne, soe kinne, ja.
Terwijl dus temperatuerferleegjend pynstillend net, uh, toe, no bin ik spontaan it wurd kwyt.
Je wurde der net better fan, it bestriidt allinnich de symptoamen sis mar.
Ja, presys, it is net ontstekingsremmend. Dat is it net.
Nee, nee, oké, nee.
Uh, en de pineholle, dat sakket al wol wat ôf?
No ja, troch dy parasetamol, mar oars net hear.
Nee, dat is wol draachber?
Ja, mei dy piltsjes, ja. Ja.
Oké, dan, wat soene je jaan de pine, in sifer? Ien is niks, tsien is alles?
No ja, it is wol bytiden sân, acht, hear. Dat is echt grut, ja.
Dat is mei dy parasetamol sa?

Gelokkich, nee, gelokkich mar. Hé, je sizze ek, je hoastje hiel bot.

Ja, dat soe miskien wol, ha ik noch net dien, ha ik noch net probearre, nee.
Nee, uh, hoastdrankjes kinne we dwaan, mar je hawwe ek sûkersykte sjoch ik. Soe ik wol foarsichtjes mei wêze want je sûkers kin der ek fan 'e mik reitsje. Want der sit natuerlik in hiele protte sûker yn hoastdrank. Uh. Jo kinne ek tee mei huning nimme, sitte we mei itselde punt, ek mei de sûker, mar huning dat werkt op ien of oare manier hiel goed tsjin fêstsittende hoast. Hoe't dat sit, ha se noch net bewezen, mar it helpt wol hiel goed.
Kinne we probearje, ja. Oké.

Uh, ja, seker. As je dan, hè, as it dan fielt dat it fêstsit en dan gean je ek hoastje hè, dan hoastje je inderdaad allegear slym op, ja.
En watfoar kleur hat dat slym? Is dat gewoan giel-grienich, of?
Nee, dat is gewoan, dat hat de normale kleur fan slym.
Oké. Sit gjin bloed trochhinne?
Nee, sit gjin bloed trochhinne, nee.
Nee. Mocht it wol sa wêze, dan is it altyd reden om te beljen namelijk.
Ja, begryp ik, ja.
Uh, en ik hear je foaral ek hiel bot oer de spieren, uh, it hiele lichem docht dus sear. Mar ha je ek mear lêst tusken de skouderblêden, of foaral spierpine?
Nee, echt, ja, troch it hiele lichem hinne. Ja.
Ja, foaral dus spierpine.

Ja, it klinkt foaral of is it op dit momint firaal. En dat betekent dat we der helaas net hiel folle oan dwaan kinne.
Oh, dat is jammer, want ik tocht fan miskien dat ik, no ja, antybioatika krije koe of sayts, hè, dat helpt dan miskien.
Kin ik my foarstelle. Nee, it is in firus en dêr helpt antybioatika net tsjin. Eigentlik, antybioatika taast ek goede dingen yn it lichem oan, bijvoorbeeld de darmfloara, dus dan sizze we, nim gjin antybioatika want dat hat gjin effekt op dy gryp. Froeger tochten minsken wol, we nimme in kuerke en in pear dagen letter is it better, mar eigentlik is dat gewoan it natuerlike beloop west.
Oké, want is der ek bijvoorbeeld, ja, is der ek in bloedûndersyk nedich? Want sjoch, ik bin ek nochris ferrekte slûch as wat. Komt dat ek fan dy gryp?
Ja, nee. Nee, net direkt. Uh. Sjoch, it komt wol fan de gryp, dy kâns is hiel grut oanwêzich, en hâldt it oan nei de gryp, in pear wike dernei, is dat altyd in reden om even te oerlizzen mei ien fan de húsartsen. Wat we eventueel wol dwaan kinne, as je tinke ik fertrou dit echt net, is dat ik even in fingerprikje doch, in CRP. Dat is foar de ontstekingswaarden, dan kinne we even útslute fan hé, is it toch net in ontsteking. Mar sa klinkt it no net. Dus eigentlik woe ik it advys jaan om eventueel fluimucil te nimmen.

Dat kinne je gewoan keapje by de drogist. Dat binne bruistabletten, dy moatte je moarns yn wetter oplosse. En dy helpt om de fêstsittende hoast ek los te krijen.

Ja, en it lukt wol gewoan om in bytsje jo daaglikse dingen te dwaan? Je kinne noch wol treprinne?

Nee, ik soe sizze, nim fluimucil, no, eventueel wat huning yn 'e tee dus. Stel, it giet oer in kribelhoast, kinne je ek noch sizze fan ik sûgje op in dropke of yts, om dy prikkel te dempen.
Oh ja. Ja, no dat is no net sa, mar oké, dat is in goede tip. Ja.

Oeh, dat is hiel ferfelend, ja.
Dus uh, dat is wol yts om rekkening mei te hâlden. Uh. Ja, dat is it foaral eigentlik.

Nee, ik ha net in wûndermiddeltsje op dit momint.
Nee, nee.
Spitigernôch net.

Dus foaral rêstich oan, nim de tiid, lústerje nei it lichem, gean net oer de grinzen hinne. Nim parasetamol, uh, fluimucil, sa't ik sis. Stel, it nimt wol hiel bot ta of jo begjinne bloed op te hoastjen, krije je lêst tusken de skouderblêden yn, sa dusdanig benaud dat je net mear treprinne kinne of in piipjende ademhaling ha, dat is altyd reden foar kontakt.

Tankewol.